En uh, no ja, it eigentlik al in dei as trije oan 'e gong dus langer as dat ik eigentlik ea gryp hân ha. En de klachten binne ek folle mear as dat ik oars oait hân ha. Uh, ik ha it wolris faker hân, mar wat ik sis, de pineholle is no folle slimmer, de koarts is folle heger, want ik ha in koarts fan achtentritich punt seis, ha ik juster metten, en dat is eigentlik heger as dat ik oait hân ha.

Ja, ja. No moat ik sizze dat it yn it begjin noch net sa slim wie, mar no ja, sa as juster, wie it sa slim dat ik echt tocht, oh, no moat ik de temperatuer ek mar ris opnimme. Achtentritich seis wie dat, ja.

Uh, no, earst, dat wie, no, in dei as trije lyn dus, dat wie, no ja, pineholle en foaral ek, ja, wurch. De hiele tiid wurch en dat je ek tinke fan no, ik ha noch wol bêst sliept mar dat je oerdeis noch iedere kear, hè, dat je it idee ha fan nee, ik bin heal, wurch, slûch. En, no ja, in pineholle dy't dus net minder wurdt, mar oanboazet. En dat wie juster dus echt foar my, ja, sinjaal om temperatuer te mjitten en belje en hjoed te sjen, ja, fan no ja, is antybioatika mooglik, of is der wat oars mooglik om der wat oan te dwaan. It duorret my no lang genôch.

Uh, ja, mar net sa bot. Nee, net sa bot. Wol spierpine, it hiele liif troch, dus dat je ek sa oeral fiele, no ja, dat it lûkt en dat it stiif is, dat it sear docht. Dat wol, ja.

Ja, dêr ha ik gjin problemen mei. Nee, dat is gjin inkeld probleem, nee.
Mocht dat nammentlik sa wêze, dan
Ja, dêr is gjin probleem mei, nee. Nee. Oké.
en dat is gewoan foaral it ferfelende. En uh, eventuele oare klachten, lykas hoastjen bijvoorbeeld?
Nee, net bot, nee, nee. It is echt dy spierpine dus, sa't ik sei, en foaral dy pineholle dy't ik echt, no ja, juster wie dy hiel slim, ja.

Uh, ik ha natuerlik wol wat aspiryntsjes nommen, want ja, dat nimme je as je pineholle hawwe. En dêrmei ûnderdruk ik it ek wol wat, mar ja, dan fiele je je wol sa slop en heal dus dat is neat wurdich, ja.
En de aspirine, helpt dat wol wat?
Uh, no ik tink dat ik juster seker wol seis of sân hân ha.
Oké, en dat is dan ferdield oer de dei?

Dan is it advys, in tip fan myn kant, nim fjouwer kear deis twa parasetamol, dan Dus dat is sowieso in tip.

Nee, dus it is net sa dat ik mei antybioatika, hè, dêr fluch in ein oan krije kin.